en dan soe ik sizze, gean los.

Uh, ja, no ik ha wat lêst fan myn foet. Se binne wat, ik ha der pine yn en wurgens en no ek al in tiid.

Nee, echt in oantal maanden, en ik ha it foaral, no ja, ik wurkje ek yn 'e hoareka dus ik rin in soad.

Ja, en makket net út watfoar skuon oftst draachst?
Uh, nee, ja. Sjoch, mei wurk ha ik wol goeie skuon.
Platte skuon, rinst net in protte op hakken?
Nee, nee. Dat yn prinsipe net.
Oké, en kinst ek wat sjen oan 'e bûtenkant fan 'e foet.

En it is ien foet of binne it beide fuotten?

Beide fuotten, ja.
Ja. Ja.
En uh, hasto alris soaltsjes probearre?

Mar ik ha der gewoan wol in soad lêst fan.
Ja. En hiest dy sels oanskaft, dy soaltsjes? Of hast dat fia de podolooch dien?
Nee, dy ha ik sels oanskaft toen inderdaad.
Hè, want op sich is dat ek noch in hiele goeie opsje om ris even langs de podolooch te gean. Dy kin namelijk hiel goed, no ja, alles mjitte en besjen. En dy kin dan de druk, en fanút dêr kinne se dy fêst hiel goed helpe.
Oké, dus dat soe dan helpe kinne.
Ja, ik tink net datst fuort uh, nei ús ta hoechst.

Dus ik tocht fan miskien hat it dêr ek noch wol ferbân mei, of net.

Ja, ja. No, dat stiet dêr op sich bûten.

Ja, ja hear, ja. It klinkt in bytsje oftst in bytsje trochsakte fuotten hast, hè?
Ja, ja, sa.
Hast noch wol in holte ûnder dyn foet?

Dat kin ek in bytsje in rol meispylje, ja seker, ja. Ja.

Oké. En tot oan dy tiid, hè, want ik, ja, wurkjen wurdt natuerlik ek lêstiger of steeds lêstiger, mar kin ik ek wat dwaan?

Ja, dat meist nimme, as dat foar dy helpt, is dat prima. Ja hear, dan mei dat wol. Mar uh, ik tink echt dat in soaltsje dy hiel folle ferlichting jaan kin en dan echt in oanpast soaltsje.
Ja, sa. Ja, ja. En dan schoeisel makket fierder net út, sis mar.
Moatst net op hakjes rinnen gean. Nee, goeie, stevige skuon. Hè, dy't goed dyn foet omslute.

Dat is belangryk.

Net slappe, dus fiterskuon is it bêste.

Dy kinst moai oansnoere.

Dêr kinst wol wat mei.

No, en komst der net út, dan bist natuerlik altyd wer wolkom om terug te beljen.